No, goeiemiddei. Ik hie begrepen dat jo hjir kamen fanwegen jo dochter?
Ja, dat kloppet. Hè, ik ha har, no ja, se is hjir by ús. Ik tink, we moatte mar nei de dokter, want ik tink dat it no in wike lyn wie, dat se yniens allegear, ja, reade bultsjes krige, eigentlik oer har hiele lichem en ja, it is eigentlik allinnich mar slimmer wurden. It wurde der allinnich mar mear en ja, ik sit te tinken fan wat kin dit wêze? Se hat der ek wol lêst fan, dus dat is de reden.

Ja, ik tink dat dat hat miskien in wike lyn ûngefear west? Dat we seagen fan hé, se krijt ynienen ja, oeral wat reade plakken.
Oké. En is dat op in bepaalde, is dat op in bepaald plak is dat ûntstien?
It siet earst foaral yn har gesicht. En no sit it eigentlik

Ja, ja. It sit no oeral.
En hoe grut binne dy bultsjes?
Uh, ja, se binne, no ja, se binne net hiel grut, it binne echt puntsjes eigentlik en it jokket hiel erch. Uh, ja.
En it jokket hiel erch seist. Is it ek pynlik?
Uh, ja. Se hat ek lêst fan koarts en ja, se wurdt gewoan, se jokket der de hiele tiid oan en it binne echt blaaskes, dus it docht har ek sear.

Mar se hie it juster, hie se it ek al en toen wie it noch wat heger, dus it, ja, it wurdt wol better, mar se hat noch steeds koarts.
Ja, dus om it even samen te vatten, hat se dus in protte, se hat dus blaaskes, dy binne ûntstien op 'e hûd, op it gesicht, en no hat se sinds twa dagen, hat se ek, ek koarts derby.

Ja, en dêrfoar fielde se har ek al min, hear, mar no wie ek echt de temperatuer heech.

Uh, ja. Dat wie wol yts wat op de, ja, by har op skoalle wienen der wol wat mear dy't hjir ek lêst fan hienen, dus ja.
En is se foar de rêst noch, want se hat wol koarts, mar boartet se noch? Iten en drinken, giet dat noch goed?
Uh, no, uh, dat probearje we wol, mar we ha wol yn 'e gaten dat se net sa'n soad poept. te iten en te drinken en ja, se fielt har ek gewoan siik, dus se hat gjin sin oan iten en drinken en se hat no ek al in pear dagen net nei skoalle west, want it is gewoan min.
Nee, presys. Ja, dat begryp ik. No, dan woe ik jo, woe ik jo dochter noch wol even besjen. En dan sil ik even sjen. No, dan sjoch ik even nei de plakjes by wize fan.

Ja, wat jo faak sjogge, is dat faak op 'e, no ja, op berneleeftiid, dat eigentlik al de measte bern it eigentlik allegear krije. En, no ja, wetterpokken binne ek behoarlik besmetlik en dus wat jo sjogge, dat eigentlik twa dagen foardat de wetterpokken uh, eigentlik sichtber wurde, binne bern al besmetlik. Dus wierskynlik hat se it gewoan fia skoalle of fia de opfang of ja, hat se it dêr wierskynlik oprûn. Uh, dus ja, ik fermoed dat dat it is.
En ja, is dat hiel slim? Want ja.
Nee, dat is eigentlik totaal net slim, uh, dus eigentlik, ja, it is in bernesykte dy't eigentlik alle bern wol trochmeitsje, de measten. Uh, ik wit net oft jo bekend binne mei bijvoorbeeld herpesfirussen?

De wetterpokken is eigentlik in soart fariant fan de herpesfirussen. Uh, dus itselde as bijvoorbeeld in soart koartsblier, dy sjogge je ek wolris. Uh, no, dit is eigentlik, sa'n soartgelyk type, uh, firus.

Uh, en dat firus kin uh, ja, is eigentlik frij ûnskuldich. Watst sjochst, is dat bern der inderdaad wolris koarts by krije of uh, dat se der wolris wat siik en wat hingerich fan wurde.

Oké.
Uh, en it is foaral, ja, foaral erch belangryk dat se der sa weinich mooglik oan jokje.

En ha jo dêr dan ek yts foar? In salve ofsa? Want ja, se is noch mar seis, dus ja, we kinne wol sizze fan do meist der net oan jokje, mar.
Ja, wat jo dwaan kinne bijvoorbeeld is yn elk gefal de nagels goed koartknippe, dat se, as se jokje, dat se minder gau, dat se it minder gau iepen klauwe.

Uh, en eventueel kinst it ek wat yndrûgje mei bijvoorbeeld uh, wat sinksalve ofsa, datst it in bytsje, ja, datst it toch probearrest om it in bytsje.
Te kalmearjen ofsa.
Te kalmearjen inderdaad en wat yn te drûgjen.

En foar de rêst mei se, kin se yn prinsipe alles dwaan. Se mei ek gewoan wol yn bad en dat soart dingen, dus dat is allegear wol, dat is gewoan goed. It kin wol wêze dat se bijvoorbeeld op skoalle of op de opfang, dat se dêr wol oare regels ha, dat se dêr sizze fan ja, wy wolle bern mei wetterpokken toch leaver net hâlde. Mar yn prinsipe, omdat der ek mear bern binne yn 'e omgeving dy't dit al hân ha. Uh, en ek omdat it faak twa dagen fan te foarren al besmetlik is, dan sizze we dat de measte, dat de bern eigentlik gewoan wer nei skoalle kinne.
Oké, dus se mei gewoan nei skoalle.
Ja, yn prinsipe wol, tenzij dat de skoalle dus oars oanjout. Dus dat soene jo even miskien even by de juf of meester ynformearje moatte.
Ja. En ja, jo sienen, it is in bernesykte, in hiel soad bern krije it, mar se hat it dan no. Uh, ja, hoe lang duorret dit, foardat it wer oer is?
Ja, faak dus, it ferskilt in bytsje. Uh, hoe snel oft dy blaaskes yndrûgje, mar faak is it wol, no ja, rûn in wike as twa wurdt it eigentlik wol better.

Uh, en wat se no ek hat mei de koarts, dat is wol yts om even noch skerp op te wêzen. Mocht dy koarts noch hiel erch oanhâlde, uh, mar jim meie as se koarts hat yn elk gefal wol begjinne mei parasetamol.

Of desnoads in zetpil, as dat better is.

Uh, mar yn prinsipe soe dat wol oergean moatte. Mocht it no echt wêze dat se echt hege koarts krijt, dan moatte jo wol echt even wer kontakt opnimme.

Uh, ja, meastal is it eigentlik in ienmalich, is it eigentlik yts datst ienmalich trochmakkest. It gebeurt hiel zelden dat bern it meardere kearen krije. Dat gebeurt faak as se, ja, faak is der dan wol wat mis dat se net goed, ja, ymmunisearre binne om ien of oare reden. Uh, mar oer it algemien gebeurt dat eigentlik noait.

En hawwe myn man en ik dan ek no noch in risiko, dat wy it ek krije? Ik ha it sels froeger wol hân, mar.

Dus nee, yn prinsipe, uh, binne jo dan net, binne jo dan net mear foar de wetterpokken.

Nee, dat makket eigentlik niks út. As se, it iennige wat echt belangryk is, is dat se yn ieder gefal goed iten bliuwt, of yn ieder gefal goed drinken bliuwt. Sjoch, as se wat minder yt foar in pear dagen, dat is net sa slim. Uh, mar as se yn elk gefal mar goed drinken bliuwt en net, dat se net útdrûget, want dat is eigentlik it grutste, ja, it meast fan belang.
Ja, oké. Dan sille we dêr goed op lette. No ja, ik tink dat we dan no genôch witte. We witte yn ieder gefal wat it is en we keapje dus de sinksalve en ja, dan wachtsje we mar gewoan ôf oft it better wurdt.
No, helemaal goed. Dan dogge we it sa. Hienen jo fierder noch fragen?
Uh, no ja, ik tink foaral, we hawwe dan noch in bern, berntsje, uh, ja, dy is trije. Rint dy dan no ek it risiko dat dy it krijt?

Mar uh, ek oansjoen, ja, oansjoen jo it al, omdat se dêrfoar dus eigentlik ek al besmetlik west is, soe it dus bêst kinne dat it, no ja, dat de broerkes en suskes it yn dit gefal ek krijen gean as se it noch net hân ha.

Foardiel is wol dat jo der dêrnei by alle bern yn ien kear ôf binne.
Ja, dat is ek sa.
En jo ha gjin, jo ha gjin baby's mear thús nim ik oan?
Nee, nee.

Dat is it iennige wêr't it wolris, no ja, wêr't we it wol goed yn 'e gaten hâlde is by echte jonge bern sis mar, minder as in healjier.

Dêr moatte we der altyd in bytsje ekstra om tinke, mar as dat net oan 'e oarder is.

Nee, net oan 'e oarder. Oké, no, bedankt.
No, helemaal goed, dan dogge we it sa.
Ja, dankewol.